Oh.

No, wat moai dat ik even by jo thús bin, Pyt.

Uh, mar wat foaral in probleem is, is dat myn knibbels, myn fingers en myn teannen, dy binne hiel swier en ek bêst wol pynlik eigentlik.
En wannear binne se dan pynlik? As je krekt fan bêd komme? Of middeis? Of eigentlik de hiele dei wol, of jûns, as je op bêd geane?
Ja, uh, eigentlik altyd wol.